Goeie.
Agoeie.
Uh, wat bringt jo hjir hjoed?
Ja, ik ha sa'n lêst fan it skouder. It is, it fielt raar en sear. Uh, ja, it is ek, it is wat waarm en read en opswollen. En uh, no, ik wit gewoan eigentlik net fan wat der oan 'e hân is, fan ja, is er dan, is it skouder dan út 'e kom? Of is der wat oars oan 'e hân? Ik, ik snap net wat it is.
Nee, nee, dat snap ik. Dêrom
It is oan it rjochterskouder, ja.

Oké, dus it is twa wiken lyn al begûn mei de klachten. Wie it toen fuortendalik al sa erch? Is it slimmer wurden yn 'e rin fan 'e tiid?
Ja, uh, ja, no ja. Dat wit ik eigentlik net. Nee. Nee, it is, nee, dat wit ik net.
Yn ieder gefal net dat jo murken hawwe.

En kinne jo it ek in plak jaan? Wat ha jo, as jo no wer ris even yn 'e holle neigean, wat ha jo yn 'e dagen dêrfoar dien? Foardat de klachten begûnen.
Ja, ik, ja. No, ik ha wol, uh, in protte dien de lêste tiid en inderdaad wat uh, foardat it begûn, ha ik ek noch even holpen mei ferhúzjen fan freonen, ja.
Oké. Ja, en normaal sprutsen uh, dogge jo burowurk neffens my? Hè, as dat kloppet yn it dossier.

Altyd mar achter it skerm sitte en altyd mar achter kompjûter en altyd mar oan it buro, ja.

Dat wie wol sa, ja. Dat wie wol sa, seker, ja.
Ja, ja. En as ik no, want as ik nei jo skouder sjoch, dan moat ik him ek even besjen. Dus dan kinne jo miskien it blûske wol even losdwaan en dan

Ja. Ja, no, dan sit ik no even oan jo skouder.

Mei dat?

Oeh, ja. Dat docht wol sear ja.
Ja. Want ik fiel inderdaad ek dat er wat read is, hè, of ik sjoch dat er wat read is en ik fiel dat er in bytsje wat dikker is as jo oare skouder, dat sjoch ik ek.
Ja, want ik ha it echt mar oan ien kant hear, de oare kant docht net sear. Nee.
En as, as jo de earm omheech dogge. Wolle jo dat ris foar my dwaan?
Ja. No, dat fielt ek net al te lekker, nee.
Nee, dat nee, ik sjoch ek dat as jo wer sitten gean, dat jo him it leafst wat tichtby jo hâlde. Dat fielt it noflikst.
Ja, ja, lekker sa smûk tsjin my oan, ja.
No, dan seine jo krekt tsjin my fan ik wol graach witte oft it skouder út 'e kom is.

No, it skouder is net út 'e kom.
Oké, no gelokkich, dat is fijn.

Dat jo hjir fuort op 'e stoepe stean.

Dan wachtsje jo net in oantal dagen. Hè, ik sjoch it ek net. Hè, in skouder út 'e kom, jo kinne dat eigentlik fergelykje mei dat jo uh, no, dat dy ergens útprikt, hè, dus op it momint dat dat skouder, hè, dat dat der útprikt, dan sjogge jo dat ek, en dan sit dêr gewoan ek in bobbel.
Ja. Oh sa, ja, datst it echt sjen kinst. Oh ja.
Ja, hy sit der gewoan echt letterlik neist.

Dat sjoch ik net by jo.

Ik fiel it net. Dus dat falt ta.
Ja. Nee, dat is. Mar ja, ik wol wol graach witte wat der dan, ja, wat wol oan 'e hân is ensa. Fan ja, sit it dan yn 'e spieren of de pezen of? Of sit it dan yn 'e botten of ja, der gebeurt ek fan alles yn sa'n skouder, mar uh.
Ja, ja. Dat snap ik.
Ja, of is it de leeftiid, of ja. Ik snap it net sa goed.
Nee, dat snap ik, dat jo dat net sa goed noch snappe. No, ik tink sels, want ha jo al, noch eventsjes trochfreegje, ha jo al, ha jo al wat tsjin 'e pine hân? Ha jo sels al wat nommen?
Nee, ik woe ek wol even witte oft dat wol kin ensa. Kin ik dat samar dwaan, ik tink fan, as der noch ûndersyk wurde moat, ik tink ja, dan as ik dat ding nim, dan is it miskien net mear hielendal goed om de diagnoaze te stellen.

Ja, ja. Nee, kloppet.
En kin it tot in bepaalde hichte? Of kinne je ek gewoan helemaal nei boven mei de earm?
Nee, no net fierder as sa hear.

Fierder kom ik net.
Nee. En as jo dan de pine omskriuwe meie, tusken tsien. Nul is ja, ik ha noait lêst en tsien is no, dan skreauw ik it út fan 'e pine.
No, dan tink ik tusken de seis en de sân ofsa? Sa wat? Ja, in stik as sân. Ja, ik skreauw it net út. Mar we binne ek noarderlingen, dus nee, we stelle ús net oan. Mar it is, ja, it is gewoan hiel, de hiele tiid eigentlik, it seurt en docht en. Dus it is net sa'n stekkende pine, mar mear, it seurt, it seurt de hiele tiid sa.

Oh. Ah, oké.

En uh, waarskijnlik toch wat troch de ekstreme belêsting troch it ferhúzjen.
Ja, dat toch, is it no toch dat ferhúzjen?

Dat fermoed ik toch wol.
No, dat is toch net bêst dat dat ek al net mear kin, hè.

Mar is dit dan slim? Is dat dan?
Ja, eigentlik is it gewoan oerbelêsting.

It is gewoan even in stikje oerbelêsting op dat stuit. Ja, dat is foaral hiel ferfelend. It is fierder net gefaarlik, it is net uh, uh.

Ja. Ja. Ja, dus eigentlik.
Kin dat dan mei medisinen?
Nee, yn prinsipe kin it net mei medisinen. Hè, jo kinne wol parasetamol nimme.
Ja, wol tsjin de pine dus.
Tsjin de pine en dat meie je ek echt wol op de maksimale doasis uh nimme, hè.
Oh, dat is wol lekker.
Dus echt fjouwer kear deis en dan twa, hè, tûzen milligram nimme. Soargje wol dat der genôch tiid tusken sit.

Ja en uh, dus dat mei. En uh, no, wat jo, want it is wol foaral in ferfelende, pynlike kwaal. It is net gefaarlik, it is net uh, it moat in soad tiid ha. Hè, dus it kin echt wol tusken de trije tot acht wiken uh duorje, foardat jo tinke fan oh ja, no uh.

Kin dat ek helpe?

Oh, no, dan gean ik dêr seker ek hinne. Oké.
Ja, de fysioterapeut kin op sich noch wol in hiel goed oefenskema mei jo opstelle. Hè, wêryn oft jo ek leare, want it is wol belangryk om toch jo gewoane dingen dwaan te bliuwen. Hè, as yts even bot sear docht, ha jo toch faak wat, no, wolle jo dat wat ûntsjen.

Nee, nee. Eigentlik is it alderbêste om safolle mooglik jo gewoane dingen te dwaan, hè, sa as jo it oars ek dogge, allinnich net troch de pinegrins hinne.
Oh sa. Ja.

Hè? Mei oefeningen dy't gewoan wat herstelle of befoarderje.
Ja. Hat, hat it, moat der dan fan te foarren, as ik bijvoorbeeld nei de fysioterapeut gean, noch in foto makke wurde? Is dat dan?

Nee, nee. Oh, nee. Oké. Dus dan is it gewoan, moat de fysioterapeut gewoan sjen, no ja, oan in hânfol klachten, wegen, sjocht dy dan fan no, wêr sit it.
sil dy foaral ek sjen gean wêr't jo bewegingsbeperking, wêr't dat yn sit.

En dat de bewegingen dêrtroch straks minder maklik gean.
Ja. Nee, presys. Nee, dat fielt wol sa. Dat ik tink fan it docht wol, de pine wurdt net echt erger, mar wol dat ik tink fan hé, it wurdt steeds minder beweechlik ofsa.

Dat it steeds wat stiver wurdt.
Ek wol logysk, want jo ûntsjogge toch. Yts dat pine hat, dat brûke jo minder.

Ja. En safolle mooglik toch gewoan probearje om de gewoane dingen dwaan te bliuwen.
Oh, dat is wol fijn om te witten, ja.
Ja, meitsje mar even in ôfspraak by de fysio.

Hè, der binne wol fysioterapeuten dy't echt wol spesjalisearre binne yn it skouder.
Oh ja? Oh, dat wist ik net.
Ja, dat kinne jo aanst wol even by de assistinte wol even oanfreegje. Hè, tiid foar brûke sis mar. No, en dan moat it tiid ha.